Ja, ja, ik ha dat wol faker hear en dat is noait sa slim, mar ik bin no, ja, minsken sizze trije wiken en dan moat it klear wêze, mar ik bin no toch al twa maand ûnderweis. Ik wit net wat der allegear oan 'e hân is.
Dat is inderdaad wol wat langer dan normaal. Uh, ha jo ek, kinne jo de pine in bytsje omskriuwe? Is it in stekkende pine, is it in seurende pine?
It is in seurende pine. It bliuwt mar hingjen en as ik dan in dei op bêd ha lein, want ja, soms is de rêst ek wol wer better, dan bliuwt it toch mar wer trochgean en ik, ik wit it net.
Nee, snap ik. Mar wat ik al wol fêst even sizze wol, is dat te folle stilstean makket de spieren stiif. Dus it klinkt hiel nuver, do hast lêst fan 'e rêch, mar it is wol tûk om te bliuwe bewegen, want dat hâldt de spieren soepel en dan ferstiivje se net.

Dus it is tidens it hurddraven is it yn ien kear
Ja, it wie gewoan mis, ik ha it lêste stikje nei hûs ta strompele.
Ha jo jo toen ferstapt? Ha jo uh?
Nee, ik ha gjin idee, ik wie gewoan op 'e dyk oan it rinnen, dus it sil net echt, gewoan, rjochtút, niks oan 'e hân, de fêste rûte.

Ja, yn ien kear klapte it deryn en ik kin niks mear. En dat ha ik wolris faker hân, dan tink ik no, dan is it even in pear dagen en dan is it klear, mar it bliuwt no mar trochgean.
En wat is de eksakte lokaasje? Sit it heger op 'e rêch, sit it leger op 'e rêch?
No, it sit yn it midden, kin dat? Ja, it is ek net heech, it is net leech, it sit yn it midden en it bliuwt mar trochgean.
Dus as we de rêch pakke, dan sit it dus in bytsje hjirre?
Ja. Ja, presys.
Dus krekt in bytsje ûnderrêch, eigentlik.
Wat kin ik hjirmei dwaan? En kin ik ek pynstillers ofsa krije, of yts wat my yn ieder gefal de spieren loshellet? Ik ha no alles al probearre, de waarmtepleisters, it sliepen, it bad, niks wurket.
Nee? Oh, dat is, ja, wêr't we sawiesa mei gean begjinne, is it, is parasetamol. Trije maal daags tûzen milligram meie jo dêrfan ha, eltse acht oeren. En as dat net goed komt, dan meie jo dêrby ek noch ibuprofen nimme, dat is krekt wer, dy meist ek tagelyk nimme. En foar de langduerichheid sille we der ek in magebeskermer by jaan, mar mei ik, seinen je al, de parasetamol slagget al net mear?
Nee, nee. Dat is echt helemaal niks. Witst, ik bliuw mar beuzich, ik ha mysels al siik meld fan myn wurk, want ik kin net iens mear sitte. Dat is gewoan in drama. Mar kin ik wol wurkje dan hjirmei? Ik snap der niks.
Dêr kinst inderdaad wol mei wurkje noch, allinnich ja, de pine is natuerlik wol hiel nuver. Mar it is wol mooglik om noch wol te bliuwe wurkjen. En faak is it miskien in idee, want as jo rjochtop stean, ha jo dan mear of minder lêst as sitte?
It bliuwt gelikens.

Nee, it bliuwt likens, it feroaret gewoan net, it bliuwt mar trochgean. Kin der ek wat oars achter sitte? Kin ik bijvoorbeeld in wervel fersketten ha? Kin it in hernia wêze? Kin it, ik lês safolle dingen op ynternet, datst it gewoan helemaal net mear snapst.
Uh, dêrfoar sille wy, om bijvoorbeeld in hernia út te sluten of oare, dan sille we der in foto fan meitsje moatte. Ha jo ek yn it ferline ek wolris earder lêst hân fan 'e rêch? Of is dit echt de earste kear dat jo oait der lêst fan ha?
Ik ha der wolris lêst fan hân, mar dan is it gewoan stiif en dan is it nei trije dagen wer klear, witst. Ik ha it noch noait sa slim hân. Dit is wol echt ekstreem.
Even sjen, jo ha ek net uh, in ferleden mei bijvoorbeeld in skeve, skeef bekken? Of?

Ja, der binne wol dingen wat jo al seinen, in hernia is in mooglikheid of in slipped disk, dan is de wervel even fersketten. Dat binne mooglikheden en dy kinne wy allinnich mar útslute wannear't wy foto's meitsje fan de rêch. En yn dit gefal is it wol tûk om dêr wol in ôfspraak foar te meitsjen, omdat it al moannen en moannen sa is en net fierder, en ek gjin inkelde foarm fan progresje yn sit, fan better wurden.

Dat mei, dat kin allegear noch wol, ja, ik moat miskien wol sizze, as jo uh, hiel folle lêst derfan krije, uh, soe ik wol altyd net stil gean sitte, ik soe faak, ik wit net watfoar wurk jo dogge, dogge jo folle sittend wurk? Of binne jo mear oan it wandeljen tidens it wurk?
Nee, ik bin wol oan it sitten, mar ik moat ek wolris ergens hinne, dus ja, it is eigentlik beide, mar ik sit mear hear. Ik bin sa'n soart kantoarmyp sis mar. Niks oan.
It is wol folle mear sitten dan datst ek.

Wat ik dan wol advisearje kin, is wol te bliuwe bewegen. Klinkt hiel tegenstrijdig ast lêst fan 'e rêch, dan moatst bliuwe bewege, dat hâldt de spieren lekker soepel, want ast de hiele tiid bliuwst sitten, dan stivest op. En dat makket it allinnich mar, soarget dat it sear docht. En wêr't men ek goed op lette moat, postuer goed hâlde, net as in âld froutsje sa gean rinne, mar gewoan.
Krekt in rollator. No, sa fiel ik my al.
Ja, inderdaad, it moat wol wêze, sa'n goed mooglik postuer te ha, want as jo in frjemde hâlding oannimme, dy kin fijn wêze, allinnich dat kin der ek foar soargje dat dy, datst wol in fergroeiïng dan krijst yn 'e rêch.
Oké, wat kin ik mear dwaan? As ik no net oan al dy medisinen wol en en al dy oare binde, wat soe noch in mooglikheid wêze?
Uh, waarm hâlde. Want waarmte hâldt de spieren ek soepel. En wat ek noch wol we sille earst even sjen wat der út de röntgenfoto's komt, want dan kinne we fanút dêrút kinne wy dan in grutter plan meitsje fan wat gean wy no eksakt dwaan. Want ja, as it in hernia is, ja, dat uh, kin wêze dat we dat mei in operaasje wer uh, hele moatte of dat wy, of dat it troch rêst toch wer goed komt, toch wer goed komme moat. Ha jo ek noch oare fragen?

Uh, fierder, ja, hoe erch is dy pine dy't jo eigentlik ha? Is dy noch wol draachlik mei de parasetamol?
Draachlik mei parasetamol. Mar ja, ik ha soms it idee dat ik gewoan stoned rûnrin.
Slikke jo dan no ek noch mear neist de parasetamol?

Oké. Uh, ja, dan soe ik wol advisearje, bliuwe bewege en pynstillers, bliuw it wol byslikken. As de parasetamol echt net goed wurket, is ibuprofen ek noch yts wat jo derby nimme meie, mar wat ik dan ek, omdat jo al langere tiid dy parasetamol, wol ik der ek in magebeskermer bydwaan, want it is net, de mage hâldt der net sa folle fan. Ast hiel lang parasetamol pynstillers slikst. En oars krije we der wol narichheid by en dat wolle we ek net.

It is ek goedkeaper gewoan by de Kruidvat, eigen merk, wurket allegear itselde.

It ienige dat der wol is, de magebeskermer, dy krije jo op resept.

Uh, fierder noch oare fragen?
Nee, we moatte earst mar dit proses opstarte en dan mar sjen, ik meld my wol wer wannear't it net mear giet.
No, goed. No, dan helpe we jo der wer fierder mei.
No, dat hoopje ik ek, tankewol.